Ja, sa ûnnoazel, sa ûnnoazel.
Witte jo noch hoe't dat bard is?
Ja, ik stie op 'e steiger, ik bin skilder en ik gie omheech, mar ja we sitte yn it fiadukt, even net yn 'e gaten dat dat beton is. Dus dat die wol hiel sear.

No, folgens my wie ik oan it skilderjen, ik doch net oars as ik oan it wurk bin. Mar ik wit it net hielendal seker. Dan moat ik, dat moat ik degenen om my hinne freegje, oft ik gekke dingen ha dien.
Uh, net allinnich, it giet der foarnaamlik om, kinne jo ek neidat jo de holle stjitten ha, kinne jo noch herinnerje wat dêrnei allegear gebeurd is? Yn de trije oeren dêrnei?
Pfoe, no, ik bin wat min west en ik ha wat dellein, dat ha se my ferteld, ik wit dat ik thús bin kaam, mar dêr falt it ek wol wat mei.

Nee, ik ha spuid en ik wie hiel draaierich, dat is eigentlik it iennige dat ik ha dien en wat ik ek wit, dat spuien, foarnaamlik dat. Ik fielde my echt net goed.
wie it gelyk dêrnei, it spuien?
Ja, dat is echt dêrnei gebeurd.
En is it dêrnei ek noch meardere kearen gebeurd?
Ja, ik sliep ek net al te bêst en ik bin echt, pineholle kontinu en no ja, hè, ha jo wolris migrêne hân? Dêr liket it wol in bytsje op. Mar dit bliuwt, dit bliuwt mar hingjen en migrêne hâldt wol op. En it is mar min en min en it bloed en it ljocht en de pineholle, it bliuwt mar trochgean.

Ja, dat, dat hâldt mar net op, it is allinnich mar.
Dus it is konstant bleaun?
It is, it bliuwt, ja, ja, en it wol net ophâlde. En ek as ik sliep, it is, nee, it fielt net fijn dêrboppe.
As jo it ljocht yn sjogge, wat gebeurt der dan?
Ja, dan wurd ik wol echt hûnsberoerd hear. Dan kin ik echt wol hiel snel wer spuie. Dat gefoel yn ieder gefal, it gebeurt net kontinu, mar dat gefoel is der dan seker.
Oké. En it is yn 'e, sûnt it ûngefal, is it yn in wike ek net ferbettere? Yn dizze wike, is it slimmer wurden?

Wat we hjir hjoed dwaan kinne, eigentlik, de harsenskodding, dat is rêst. Dus ek, omdat ljocht ek ferfelend is, yn in donkere romte, gerdinen ticht en rêst hâlde.
En hoe lang moat ik lizzen bliuwe dan? Ik bedoel, ik moat ek wurkje.
No ja. Uh, even tinke, no, it is sawiesa in wike, allinnich wat ik op dit stuit in bytsje soargen om makke, is uh, dat jo der al in wike mei rûnrinne en it ek, en it net ferbettere is. Ha jo ek dêrnei, ha jo toen it bard is, ha jo toen ek mear rêst pakt? Of bist gewoan, binne jo gewoan trochgien?
Ik bin eigentlik gewoan trochgien.
Wat ik, wat wy yn dit gefal, wat ik yn dit gefal wol even dwaan wol, is dat we wol even in ôfspraak meitsje by it sikehûs en even in foto meitsje fan 'e holle, oft der net yts slims bard is. Dat der net in uh, skuortsje yn 'e skedel sit, of uh, dat der in lytse bloeding west is. En dan kinne we dat sawiesa útslute, dan kinne we dan fanút dêr dingen, oarsaken útslute. Mar hoe lang't dit noch duorje sil, dat doar ik net mei sekerheid te sizzen. It kin, as jo fanôf no rêst nimme, tsjustere romte en minder, ja, sa min mooglik stimulaasje en goed rêst pakke, dan kin it wêze dat it yn wike, minder dan in wike al oer is, allinnich, dat kin ik net mei sekerheid sizze. Oft it uh, in wike of twa wike is.

In skuortsje yn 'e skedel, dat moat fansels wer hele en dat is in proses dat wol in pear wike duorret, dat giet net fan de iene op de oare dei.
Mar in holle is hurd, dêr sil toch net samar in skuor yn komme?
wat jo my wol fertelle, it gie blykber goed hurd mei de holle tsjin it betoan oan bonke.
Ja, dat wie net handich.
Nee, dus. Uh, ja, fandêr wolle wy gewoan even útslute. En it wichtichste op dit stuit is rêst hâlde, tsjustere romte en ja, dat is, dat hâldt wol yn, it wol siik melden foar it wurk, allinnich, ja, dêr uh, is toch ZZP, binne jo ZZP'er? Of uh, binne jo?

Ja, mar ja, siik. We sjogge niks, hè.
Nee, we sjogge niks, mar dat is it hiele, dat is it gefaarlike. We sjogge it net, omdat it yn 'e holle sit.

Ja. It wichtichste is lekker rêst hâlde, kalm, uh, de kalmte oppakke en goed, en safolle mooglik sliepe.

Ha jo noch oare fragen?

Moai. Sille we dat dwaan en wannear't we dêr de útslach fan hawwe, dan sil ik wer kontakt opnimme mei jo.
Dogge we dat.